No, goeie.
Ja, no, dêr wie ik al wer. Ik wie der lêsten ek al, mar dêr wie ik wer. Ja, uh, ik bin eigentlik al, al sa'n twa wike siik. Dus uh, ik fiel my net goed. En ik tocht no, even op bêd en genôch sliepe en rêst, en gewoan rêstich oan dwaan, mar eigentlik is it allinnich mar slimmer wurden. Ja. Dus ja, pineholle en koarts en uh, ja, dus no ja, de lêste dagen, ja, krij ik ek lêst fan 'e kiel. Dus dan is it wat, hè, gewoan mei it slokken.

Ja hè? Ja. No ja, soms hearst it sels wat oars, as no, dan in oar it heart dan. Mar uh, ja, nee, dat fielt, fielt net fijn. En no ja, ik ha dus wol koarts en ik hie uh, no, ik ha it even metten, hè, de koarts en it wie achtentritich sân dus dat fûn ik noch wol aardich. Dat uh, en ik ha eigentlik noait koarts, dus dat fûn ik toch wol hiel raar. En ja, it duorret lang en uh, ja, no, it wurdt dus inderdaad net better, allinnich mar slimmer en dan, ja, dan komt, no, dy kiel derby en uh, ja, it is ek wol wat opset hjir, hè, dan no, it fielt wat dik.

Dus uh, no, en ik bliuw sa wurch. Dat is echt, en sliepe en uh, echt genôch sliepe. No, wol njoggen oeren per nacht, as it net mear is, mar ik bliuw hiel erch wurch en uh, no ja, ik kin eigentlik ek net mear nei it wurk no. Dus uh, werken, ja, werken wol net. Dus no ja, ik ha it wurk belle en sein fan ja, it giet net. Dus ik bin no al in wike thús, dus uh, ja. En ik bin eigentlik noait, ik meld my eigentlik noait siik foar myn wurk. Dus dat, no.

Ja, sa'n wike as twa lyn.

Ja. En wie der dêr, fan te foarren, hat dêr ek yts, hè, kamen jo thús fan fakânsje? Of uh, hat der ek yts plakfûn of?
Nee, dat soe ik net witte, ik wie gewoan lekker oan it wurk en ja.

Dus ik wol graach earst even yn jo, uh, kiel sjen.

Dus dat dogge we no even en uh, no, dat is altyd even in bytsje ferfelend, mar dan kom ik even mei sa'n, sa'n houten stokje, witte jo wol, druk ik even jo tonge in bytsje nei ûnderen en as jo dan even A sizze wolle, dan uh. Ja, no, dan fiel ik ek eventsjes by de kiel.

Dus dan tink ik wol, no, jo liif is wol oan it wurk, om it sa mar even te sizzen.
No, sa fielt it ek, ja.
Ja. Hè, jo jouwe oan, ik bin hiel wurch, ik sliep wol njoggen oeren iedere nacht.
Ja, of soms noch wol mear, ja.

Ja, eigentlik wol, ja. Ja, dat skeelt net al te folle.

Oké. No, dan wol ik toch noch een fierder ek lichaamlik ûndersyk dwaan. Dus no, meie jo wol even op 'e bank lizzen gean en dan even, it blûske even los en de broek even in bytsje nei ûnderen.
En skuon ek út?
Moai.
Ja, ik doch de skuon even út, set ik se even dêr del. Ja.
Ja, no, dan fiel ik eventsjes oan jo búk, om toch even in oantal dingen miskien even út te sluten en even te sjen hoe en wat. No, dat ha ik dan by dizze dien.
Ja, no, dat fielt net raar hear.

No, dan uh, meie jo no de klean wol wer oandwaan en dan sille we der eventsjes fierder nei sjen. Uh, no, as ik it ferhaal, ha jo sels ek ienich idee uh? Want ja, de measte pasjinten dy't hjir komme, dy hawwe al lang googele.
Ja, nee. Uh, no ja, it koe, ik ha ek al even sjoen inderdaad, even wat dingen besjoen. En natuerlik komt AI dan ek wol gau sich dermei bemuoien, mar ja, ik ha sayts fan dit binne klachten, dan kinst fan alles en noch wat ha. Mar it is wol sa fan dat, uh, dat ik betocht fan ja, in kollega hie eigentlik itselde, en dy hie it al, no, echt al wol folle langer lyn. Dy hie wol in wike as seis lyn hie dy ek fan dy klachten. En uh, dy sei úteinlik dat er, dat er de sykte fan Pfeiffer hie.

Ja, ja. No ja, jo klachten lykje wol wat dy kant op te gean, hè?
Oké, ja. Toch wol, hè?
Ja. Ik wol foar de sekerheid toch ek jo longen even lústerje, toch even hearre oft it miskien ek wol yts is dat miskien út de longen wei komt, ek omdat jo bot lêst hawwe fan 'e, fan 'e kiel.

Dus dan meie jo aanst wol even goed djip ynademje, dan kin ik dat eventsjes belústerje. Ja, no, dêr hear ik niks ôfwikend yn.
Oh, gelokkich. Ja, dat is wol fijn. Moai.
Dus dêr komt it net wei, dus ik, no, der is eigentlik mar ien manier wêrop't we derachter komme kinne, no, oft jo miskien ek de sykte fan Pfeiffer hawwe en dat is uh, bloed. Uh, hè, dat we even bloedûndersyk dwaan moatte.
Ja. Oké, no, dan moat dat, ja.
Ja, dus dêr sil ik even in formulier foar ynfolje en dan krije jo dat mei en dan moatte jo eventsjes, hè, even bloedprikke, even ôfspraak meitsje en dan komt dy útslach, dy komt wer by my.

Nee. Oké, no ja, dat, ja, dat sil dan tink ik toch wol. No ja, ja, ik wit net oft ik der no wol of net bliid mei bin. It is, ja, hoe slim is it Pfeiffer dan?
No, yn prinsipe uh, is de sykte fan Pfeiffer is natuerlik in hiele besmetlike sykte.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

Wol besmetlik, oh.
Ja, it is hiel besmetlik en no ja, dat witte de measte minsken ek wol. Hè, it wurdt natuerlik ek wol de kusjessykte neamd, hè, dus yn prinsipe wurdt natuerlik, it wurdt oerdroegen troch speeksel.

Ja, mar ja, dat witte jo net, en op sich makket dat natuerlik no ek net safolle út, want dat is, jo hawwe, no, jo sitte hjir no oan tafel. Mar it is wol goed foar josels om goed te witten, om goed de hygiëne yn acht te nimmen, hè. Dus jûns waskje.

Soargje dat jo alles, kopkes goed skjinmeitsje. No, en yn prinsipe is, is de sykte fan Pfeiffer is net hiel slim.

In hiel soad minsken krije dit firus wol, allinnich de measte minsken, dy wurde der net sa bot siik fan.

Ja, mei dy koarts en alles derby. En it duorret ek sa lang.
Ja, dat kloppet. Hè, jo, yn prinsipe moat it sa wêze dat dy pinekiel uh, uh, no, dy soe net sa hiel erch lang oan

Nee, dat soe net ferskriklik lang duorje moatte. Hè, en ha jo dêr, bliuwe jo dêr lêst fan hâlden, dan meie jo altyd ek dêrfoar parasetamol nimme.

In healjier wurch bliuwe? No, dat fyn ik toch wol hiel freeslik. Ja, no, dat is net bêst mei myn wurk ek.
Nee. No ja, dat is wol, hè, en it is ek sa.
Ik bin dêr wol, ja, no, ek wol, ik hie it wolris earder heard, mar ik fyn in healjier, no't jo it sa sizze, fyn ik toch wol hiel slim, ja.

Ja, mar de measte minsken, no, de measte minsken giet it wol wat hurder. En probearje ek wol safolle mooglik de dingen dwaan te bliuwen wat noch wol kin, hè. Want it is net sa dat de sykte fan Pfeiffer earder oergiet as jo mear sliepe of ekstra rêste of uh, dat jout niks.
Mar kin ik dan net folle dwaan dus? Want ja, hè, jo seinen fan no, tink om de kopkes ensa, mar it is úteinlik om oaren net wer te besmetten.
Ja, dat kloppet.
Mar om mysels kin ik no net safolle dwaan.
Nee, jo moatte goed sûn ite, mar dat moat natuerlik altyd gebeure. Dus goed uh, om dysels tinke, hè, der binne ek gjin medisinen foar dy't it, dy't it sneller meitsje. Dus jo moatte dit útsitte.
No, dat is wol, ja, ik sit echt even fan wat kin ik dan noch wol dwaan. Mar net safolle dus. Ja, uh, mar hoe kin it dan? Hoe ûntstiet it dan?
Ja, dat is echt in firus dat oerdroegen wurdt.

Mar kin it dan ek, dat it altyd sa bliuwt? Want hearst wol minsken dy binne dan hun leven lang wurch, hè, mei uh, mei longcovid en dat soart dingen. Kin it dan ek hielendal chronisch wurde?

Nee, komt it net wer dan?

Oké. Mar kinst, kinst wol wer opnij besmet wurde tink ik? Of net?
Ja, yn prinsipe, as jo dat firus hân hawwe, komt it net werom.
Oké, dus dan krijst it mar ien kear.

Oh. No ja, dat is dan noch wol moai, mar uh, ja. En uh, en folgens my hat in omke fan my it ek wol in kear hân, mar hast der dan ek mear kâns op? Hè, as it yn 'e famylje sit?

It is in, it is in firus. Hè, mar sa as ik sastraks al sei, de measte minsken krije eins dat firus wol.

Ja, allinnich de measte minsken wurde der net siik fan.
Nee, presys. Oh. No, dus dan ha ik wol echt pech.

Ja, dus soargje goed foar josels.

Wat ekstra fitamyntsjes.
Oh, dat doch ik al safolle, ja.

No, is goed om te witten, want ik fyn dat al te lang op bêd lizzen, wurd ik ek net echt lekkerder fan. Dus dêr wurde je ek sa stiif as in planke fan.
No, litte we earst mar eventsjes bloedprikke. Dan witte we it seker.
Ja, bêst. Ja, dogge we dat. No, dankewol.
En dan meie jo my oer twa dagen belje foar de útslach.
Dogge we dat, ja. Moai, dankewol.